Goeiedei. Ik kom krekt fan 'e húsdokter. Ik ha in pear wiken lyn dêr west, want ik hie aardich wat klachten. Ik wurd moarns wekker mei hiele stive gewrichten yn myn fuotten. Se binne read en opswollen, en ik kin eins gewoan net mear normaal funksjonearje. Bin no tydlik stoppe mei myn wurk. Ik hoopje dat it noch better wurdt, mar it docht echt in hiel soad pine. Ik hâld it gewoan net mear fol, ik bin hiel wurch. Ja, ik wit net sa goed wat ik moat. Ik ha noch gjin medisinen. De húsdokter hat my oanret om nei dy ta te gean.
Foar de fuotten.
Ja, foar de fuotten.
Ja. No, ik kin even sjen hoe't de fuotten derút sjogge. Doch dyn skuon mar út en dyn sokken. Dan sille we ris even sjen. No, ik sjoch inderdaad dat de gewrichtjes wol in bytsje opset binne en dat de fuotten waarm oanfiele en is it ek sear pynlik as ik deroan kom?
Ja, it docht hiel.
Dus dan dogge we hiel foarsichtich, en de fuotten even wat omheech sadat it bloed in bytsje weromrint en sa kin ik dan de neils foarsichtich knippe. En it ielt yn bytsje fuorthelje. no, ik soe dy dan wat advys jaan kinne fan nei de reumatolooch ta gean, dan kin dy miskien wat fierder ûndersiken dwaan fan yn hoefier oft dyn reuma is. Ik kin allinnich de soarch dwaan foar de fuotten. en ik soe it dan op priis stelle datst mei in wike of seis wer werom komst, dat we ris even wer sjogge hoe't it der dan hinne leit. En ik kin dy wat skoechadvys jaan en leefadvys, ast seist fan ik ha dêr wol earen nei, dan moatte we it dêr even oer ha.
Ja, ik wol wol hiel graach advys ha, want ik bin faak moandeis oan it sporten en dan hurddrave en dan woansdeis noch wolris swimme, en fierder bin ik folle oan it kuierjen. Mar no wurd ik elke kear sa wurch fan it sporten, dat ik it idee ha dat it hast net sûn is om te sporten, omdat ik fiel my der net fitter troch, mar ik fiel my der júst wurger troch.
No it is seker sûn en dan moatst der wol fan útgean datst ek wer goede rêst nimst en ek in goede nachtrêst, want dat is ek hiel belangryk. En no ja, fierders, fynst dysels ek te swier? Want dan soest miskien dêr wat oan dwaan kinne. Kinne. dêrfoar kinst nei in diëtiste, dat kin dokter ek foarskriuwe as er dat noch net dien hat. Dat soe ek kinne. En ik. En ik kin dy wat skoechadvys jaan, datst nei in goede skuonwinkel giest mei goede skuon mei goede sachte soalen, ik soe net te tinne soalen nimme, dus soalen datst net elke stien fielst yn 'e strjitte.
En it is no simmer, kin ik dan op bleate fuotten troch it sân rinne, en slippers oandwaan? Of soe dat net kinne?
Do meist wol op bleate fuotten troch it strân rinne lekker yn it sân, dat is allinnich mar goed, want dan joust dyn gewrichtjes, dy stimulearrest dan ek wer wat yn beweging, dus bloedtrochstreaming is altyd goed, dat it goed trochstreamt. Dus dat is allinnich mar goed.

Dat jildt ek foar sokke sporten. Goede skuon oandwaan. En, no ja, ast ek lêst hast fan de pols of fan de hannen hast, dan soest dêrfoar miskien ek beskerming oandwaan kinne.
En ha jo ek advys om de pine minder te meitsjen? Ik ha no ibuprofen probearre en parasetamol, ik probearje it no al in wike mar de pine wurdt net echt lichter.

En watfoar medisinen soe de húsarts dan foarskriuwe?
Tsjintwurdich wurdt der foaral prednison foarskreaun of methotrexaat, wat ik wit.
En dat slikst elke dei?
Dat wit ik net, hoe't dat fierder foarskreaun wurdt, dat sil ek foar elke persoan oars wêze.
Kin it wêze dat de gewrichten fan myn fuotten ea wer normaal wurde? 04:48 S: Yn prinsipe, foar safier't ik wit, dan giet reuma eigentlik noait wer oer. Dat is wol eigentlik foar it leven, dat is mei leare leven.
Dus it kin allinnich mar slimmer wurde?
It kin allinnich mar slimmer wurde, mar je kinne it in hiel skoft wol, yn dy sin, stilsette. Troch en medisinen en je leefwize en bewege. Mar je moatte de tearing nei de nearing sette, je moatte dus net te folle wolle fan je lichem en toch de balâns fine tusken wat wol kin en wat net kin.
En sil de pine minder wurde, sadat ik wer oan it wurk kin? Ha jo dêr advys oer?

Ja, dat soe in hiel goed idee wêze, dat je wat mear hinne en wer kinne, dat je ris even stean te wurkjen en ris even sitten gean kinne en ris even rinne kinne.

No, dat fiele je. Dan moatte je wer sitten gean. Dan moatte je nei je lichem lústerje en ja, bewege is goed, dus as je stilsitte, dan slaan dyn gewrichten ek earder wer fêst. En dan wurde je stiif.
Ik bin bêst wol jong, ik ken eigentlik niemand om my hinne dy't ek reuma hat, ik bin noch mar seisentweintich. Mar hoe kin it dan dat ik no yniens reuma ha, en oaren net?
Ja, dat soene je in dokter freegje moatte, hoe't dat no krekt kin. Hè, miskien, ja, is der in oare faktor. Ha je siik west, of ja, is der yts mei ien fan je organen, dat wit ik net.
Myn mem hat ek reuma, kin dat in ferbân wêze?
It is yn prinsipe, sa't ik it leard ha, net erflik, gjin erflike faktor, mar it is wol sa, yn bepaalde famyljes komt it wol faker foar.

It is wol faker dat wannear'tst mei minsken praatst, fan ja myn heit hie it ek of myn mem hie ek lêst fan reuma, mar it wurdt ek wolris wat ferward mei artritis, dat is dan âlderdomsreuma, dus ja, it is ek sa, hoe âlder oft we allegear mei elkoar wurde, hoe mear kwaaltsjes oft we krije. Hè, dus dat is sa, dus je moatte toch besykje om dêr in wei yn te finen, sadat je dêrmei leve kinne.
Want ik sil ik letter noch wol rinne kinne? Of sil it gewoan mei de tiid mei úteinlik toch sa erch wurde dat ik net mear rinne kin?

Hartstikke bêst.